Ja, ha lêst fan pine, wat stiifheid yn myn uh, rjochterheup. En it sit meastal in bytsje wat yn myn lies, de ljisk. En it strielt soms ek wol in bytsje wat út nei myn skonken en nei de knibbel.
Oh, dat is ferfelend.
Ja. Ja, en ik merk dat it mei name is as ik, ja, út 'e stoel komme moat of dat ik even in skoft stilsitten ha en dat ik dêrnei wer yn beweging komme moat. Dus dan docht it it searst. En inderdaad ek, it út bêd kommen en uh, it sliepen giet ek uh, net sa goed.
Oké. Dat klinkt allegear hiel ferfelend.

En sinds wannear ha jo dizze klachten?
Ja. No, it is elke kear is wol in bytsje wat de uh, uh, ja, ik ha elke kear wol in bytsje wat dêr lêst fan, mar dat it echt sa, sa stiif wurden is, dat is de lêste, no, pear maand tink ik.
Ja. En uh, jo sizze de rjochterheup, links ha jo helemaal gjin lêst? En dus pine yn 'e heup en stiifheid by it opstarten. En as jo dan yn 'e rin fan 'e dei sjogge, wurdt it dan minder stiif? Nimt de pine ôf? Of is it de hiele dei dat jo pine ha, stiifheid ha?
Nee, it wurdt, as ik ienkear op gong bin, dan wurdt it dus gewoan wol minder stiif, mar as ik dêrnei dan dus gewoan wer even wat sitten gean ofsa, dan uh, ja, dan ha ik der dêrnei wer lêst fan.
Ja. En ha jo de hiele dei pine? Of giet dat op en ôf?
Ja, it giet op en ôf en dat is ek in bytsje wat, ja, op in bepaald momint, dan akseptearrest ek dat it der is, dus ja, dan tinkst oh ja, god ja klear, dan gean ik gewoan wer troch.
Ja. En as jo nei de ôfrûne moanne sjogge, uh, hè, nimt de pine dan ta? Of merke jo dat it in bytsje itselde bliuwt? Of?
Ik merk wol dat it faker wurdt dat ik der lêst fan krij. En dat it ek faker is dat ik it net sizze kin, sa fan no, ik gean wol, ik fiel it mar uh, ik kin der noch wol mei omgean. Nee, it is no faker dat ik tink, ik moat no even in ibuprofen of in parasetamol nimme.

No, ik probearje se sa no en dan mar te dwaan, mar ik merk wol dat it no struktureel wurdt.
Ja. En hoe faak nimme jo dy parasetamol op in dei?
Ik probearje dat te dwaan neidat ik yn beweging, as it echt net giet, dan probearje ik it. Mar ik bin no wol safier dat ik ek tink sayts fan no ja, lit ik no mar even moarns betiid al yn te dwaan, sadat it dan maklik opstarten is.
Ja. En nimme jo dan twa tabletten fan fiifhûndert miligram of nimme jo ien?
Nee, earst ien.

Uh, ik bin begûn mei twahûndert, mar ik sit no wol op fjouwerhûndert.

Dat soe bêst kinne, ja.
Oh, oké.

Nee, nee, nee. Ik probearje safolle mooglik sûnder medisinen, want ast ienkear begjinst, dan, ik wol net sa'n bakje ha dat ik mei alle medisinen, nee. Ik probearje it noch in bytsje zelfredzaam te hâlden.
Nee, dan kin dat dêr wol fan komme inderdaad.

Ja, mar mei dy heup, wurd ik no wol in bytsje wat benaud dat it dan dus gewoan bliuwend bliuwt en dan tink ik ja, ik wit ek net helemaal wat no, ja, ik wol wer gewoan even normaal rinne kinne en fytse kinne en ja, ek minder dy medisinen brûke. Dus ja.
Want merke jo dat it jo beperkt yn jo daaglikse leven?
Ja, want ik sliep hartstikke slecht, ek allegear omdat, ja, ik kin my draai net fine nachts en oerdeis, ja, wurdst ek in bytsje wat benaud om überhaupt yts te dwaan, dan tinkst ja, as it aanst wer ris gewoan begjint te seuren, dus do wolst ek net fier fuort ergens wêze, op 'e fyts ofsa, datst tinkst no ja, ik moat aanst ek wer weromkomme kinne.
En jo sliepe net troch de pine, ha jo pine as jo op de heup lizze, of is it konstant oanwêzich?

Ja. En ha jo ek tintelingen yn 'e foet, of in dôf gefoel?
Uh, soms, mar noch net sa faak.

Ja, dat merk ik soms ek wol, mar dan tink ik dat dan elke kear fanút de heup komt, dus dan tink ik oh ja, dat is wer yts fan de heup, dus dat is.
Ja. En ha jo al fysioterapy probearre?
Ja. Dat giet dan eventsjes, se nuansearje wat en se jouwe my wat oefeningen, mar no, dan tinkst dat it dêrnei wer better giet, en dan bist it wer fergetten en dan komt it wer.
Ja.

Dus dat helpt eigentlik net.
Nee. Nee, net struktureel. Op dat momint wol.
Of dry needling of akupunktuer of yntape?
Heup yntape?

Oh. Nee, it earste wêr't ik oan tocht wie de slitaazje.

Dus noait witten datst it ek mei akupunktuer dwaan kinst.
Nee, no, ik sil even, hè, it klinkt wol as slitaazje, foaral mei dy opstartpine en stiifheid, mar ik sil de heup even ûndersykje, dus jo meie wol even de skuon en de broek útdwaan en dan meie jo op 'e bank lizzen gean en dan meie jo op 'e rêch lizze. Meie jo wol de rjochterfoet even gestrekt omheechdwaan. Hoe giet dat?
No, dit is al.
Jout dat pine?

Ja, ik fiel it hjir.
Ja, en wêr is dat?
Dat sit hjir, dus dat is presys dêr.

No, dan meie jo de foet even hingje litte, dan pak ik him even op. Dan bûgje ik him njoggentich graden en draai ik de heup even yn endo- en eksorotaasje. Uh. Uh, en dan is der by eksorotaasje pine en by endorotaasje ek. Uh, dan druk ik uh, of dan fiel ik even rûn de slymbeurs, de No, dat. De no, dat is net pynlik. Dan fiel ik yn 'e lies, ek even oan 'e pezen en oan 'e heupkop. Ja, en dêr jouwe jo toch wol in hiel soad pine oan. Jo noch even sitten gean op 'e bank en de fuotten bungelje litte, want ik wol noch wat refleksen teste. Dan test ik de kniepeesreflex, no, dy binne links en rjochts itselde. Achillespeesreflex, dy binne links en rjochts ek itselde. En de voetzoolreflex, ik kribelje even mei myn reflekshammer ûnder jo foet. No, dy binne beide plantair, of se binne ôfwikend. Uh, en dan haw ik rjochts in refleks fan Babinski. Uh, dan meie jo noch even stean gean. Uh, en dan sjoch ik nei de SI-gewrichten. No, dy stean beide op gelike hichte. Meie jo foaroerbûgje. Docht dat ek. Docht dat ek sear?
No, it is allegear wol in bytsje wat stiver as normaal.
Ja. No, as ik sjoch nei de knibbelploai, dy stean ek op gelike hichte, dus gjin verschil. En uh, ek neurologysk sjocht it der allegear goed út. Uh, ja, it klinkt wol in bytsje as heupslitaazje, dus wat ik foarstelle wol, is earst in foto meitsje litte. En dan gean we nei de, stjoer ik dy nei de röntgenôfdieling en wurdt der in foto makke en dan kinne we sjen oft dêr slitaazje is, oftewol kraakbeenferlies.
Oh, en hoe ferlies ik dat, kraakbeen?
Ja, dat is âlderdom.

Ja, dat is yn 'e rin fan it leven en we wurde steeds âlder, dan, ja, eigentlik, ja, wêr fergelykje ik it mei, dat makket ek niks út. Mar gewrichten, dêr sit wat oalje tusken. Dat is yn 'e rin fan it leven en we wurde steeds âlder, dan, ja, eigentlik, ja, wêr fergelykje ik it mei, dat makket ek niks út. mar gewrichten, dêr sit wat oalje tusken, dat is, dat is it kraakbeen mei wat floeistof, dat neame we dan synovia. Mar dat soarget derfoar dat sa'n gewricht soepel beweecht en de heupgewricht is in kop yn in kom, dus dat kin eigentlik hiel moai alle kanten út bewege, as it soepel ferrint. Mar hoe âlder oft je wurde, hoe minder floeistof oft der sit en kraakbeen, dat brokkelt ek wat ôf. Dus wat der dan gebeurt, is dat it steeds stroefer ferrint en op in gegeven momint sa weinich kraakbeen mear is, dat de kop, it bot fan de kop op it bot fan de kom terjochte komt en ja, dan begjint dat en stiif te wurden en pine te jaan.

No, mei fysioterapy wol, want wat we mei fysioterapy dogge, is spierfersterkende oefeningen faak. En hoe sterker oft dy spieren wurde, hoe minder oft dat gewricht belast wurdt, omdat dy spieren dat opfange. En in soart fan natuerlike brace foarmje. Dus dat kin en sowieso pynstilling en dan soe ik de parasetamol trije tot fjouwer kear deis en dan twa tabletten per kear, want dat wurket it bêste. En it wurket it bêste as jo in parasetamolspegel opbouwe yn it bloed en dan de ibuprofen, soe ik trije kear deis fjouwerhûndert miligram nimme en dan jou ik jo even in magebeskermer derby, want jo binne toch wol wat gefoelich foar de bywurkingen.

En kinst de ibuprofen en de parasetamol tagelikertiid, dat is folgens my datst de iene wol, dy hoechst net apart, dy kinst beide nimme?
Ja, ja, en dat fersterket mekoar eigentlik ek noch yn it pynstillende effekt. Hè, en soms dan is it ek handich om earst parasetamol en dan nei trije oeren dy ibuprofen en dan trije oeren letter wer de parasetamol, hè, dat jo it sa wat ferdiele, dat kin ek. Dus it kin op alderlei mooglike manieren.
Oké.
En ja, dan kin ik jo ek noch trochstjoere nei de orthopeed en dy sjocht dan hoe fier oft de slitaazje is en oft der in yndikaasje is om jo in heupproteze te jaan.
En foar it sliepen? Is dat dan ek, kin ik dan de pine uh, om in bytsje better te sliepen, kin ik dan ek wol goed parasetamol en ibuprofen nimme of moat der dan in slieptablet?

Oh, dat moatte we net ha.
Nee, en op in gegeven momint wurket it eigentlik helemaal net mear sa goed en dan wurde je der ôfhinklik fan en dan moatte je steeds heger dosearje en ja, we wolle net minsken yn in ferslaving terjochte komme litte.

Dus dat hat net de foarkar.
Nee, oké. Dus dan is it dus inderdaad dy syklus fan ibuprofen, parasetamol. Dat is dan ek foar it sliepen.

Hè, stel, it soe in slijmbeursontsteking wêze, dy sit mear oan de sydkant fan de heup. Ja, dan is it net lekker om dêrop te lizzen, dus dan kinne je dat it bêste vermijden, en dan soene we ek noch neist de pynstilling noch in kear in ynjeksje jaan kinne mei ontstekingsremmend middel. En dan spuitsje we mei in lange nulle, spuitsje ik wat ferdôving yn en wat ontstekingsremmend middel, corticosteroïde en dêr ha we eigentlik wol hiele goede resultaten op by in slijmbeursontsteking. Mar dêr tink ik by jo net oan.
Nee. Slitaazje dus. Oké, dus dan is it pillen, it is dus inderdaad foto's meitsje litte no en uh, gjin slieppillen.

Nee, en bewege is eigentlik hiel goed.

en as jo dan yn beweging binne, dan.

Dat sizze se fan swimmen toch ek altyd? Dat dat ek.

Ja, prima. No, dankewol.
Sukses.